Goeiemiddei. Jo binne hjir kaam omdat jo noch steeds net nei in oantal moannen uh, gewoan op 'e poat sette kinne.

Ja, dat is, dat is hiel begryplik, en dat is ek in bytsje nuver eigentlik want jo hawwe, even sjen, neffens my, minder as in moanne yn it gips lein?
Ja, ja. En no ja, ik doar gewoan net mear te rinnen. Ik wit net mear wat ik dwaan moat.
Nee, dat is hiel begryplik en dat is uh fanôf, wannear is it begûn? Dat it, want toen it brutsen wie, koe it noch wol, mar it is in dei dêrnei is it slimmer wurden? Of ha ik dat fout?
No ja, ik ha it idee, miskien kin it ek mei myn diabetes te meitsjen ha? Aangezien ik dat ek ha en ik ha der wol hiele ernstige ferhalen oer heard en ik bin no sa bang en ik, ja, ik doar it gewoan net te brûken.
Yts dat in rol spylje kin. Nee, diabetes, dat is, dat is wol yts dat in rol spylje kin yn it, yn it genêzen fan in breuk, want diabetes kin ieren oantaaste en it goed genêzen fan in botbreuk, dêr moat folle bloed nei ta, dat moat, want ja, hoe mear bloed derby komt, hoe better it genêst. En it is ek, ja, hiel erch spitich, omdat der min op 'e bonke sit, is it sawiesa al in langer proses dan normaal. Want as de bonk brutst hjir, dan is it hiel goed trochbloeden, dat heelt folle rapper en dan kinne we it ek folle better fêstsette dan as it hjir 'e midden is, dêr sit folle minder bloed. En dêrtroch is it genêzingsproses faak ek wat langer en jo hiene ek lêst fan diabetes, dat kin dat inderdaad wol beynfloedzje, mar yn hoefier ha jo lêst fan dy diabetes? Ha jo noch wol gewoan goed gefoel yn 'e teannen? Of is dat ek fermindere?
Nee, ik ha noch wol gefoel yn myn teannen, mar ik bin bang dat as ik der wat op set, wat gewicht of wat dan ek, dat it samar wer brekken giet en dat it gewoan allegear net, no ja, de pine dy hâldt dan oan en, en ja, wat moat ik dertsjin dwaan? Hoe lang duorret dit? Hoe lang bin ik hjir noch mei oan?
Normaal is in normale botbreuk is faak in kwestje fan faak seis wiken. Mar diabetes kin de boel inderdaad wol, wol beynfloedzje, wêrtroch it langer duorret, mar even sjen, dan moat ik even sjen, allinnich uh, fjouwer moannen lyn ha jo uh, de bonke brutsen en dat is wol in abnormaal, uh, lange perioade. Ek net nei in moanne it gips derôf, it noch steeds net goed kinne belêste, mar dat kin ek wêze, dat de bonke net goed tsjin elkoar oan sitten ha. Want ast in, wacht even, hasto in pinne foar my? Wannear'tst, it giet om it kútbeen, hast yn 'e poat, hast twa bonken sitten, hast de wat gruttere, dat is dyn skeen. Hast noch in oare, dy is wat tinner. dy giet der in bytsje by del, in bytsje efterlangs. En dy is hjir ergens brutsen. En it kin wêze, omdat de grutste belêster, is dizze bonke, dat is dyn skeen. Dêr komt it measte gewicht op, dizze komt folle minder gewicht op. En wat it dan wêze kin, is dat wannear't dy breuk dus ûntstien is, dat der in te grut gat tusken beide bonken sit, wêrtroch dy net goed nei elkoar ta groeie kinne. Want by normale botten, by in normale botbreuk wolle wy safolle mooglik dat dy bonken tsjin inoar oan sitte, we wolle eigentlik it belêste, datst it belêste kinst, want as der druk op dy bonken komt, dan giet de genêzing folle better. Mar omdat de grutste uh, krachtlade is dyn skeen. En wêrtroch dit folle muoiliker bynt mei elkoar wer.

Uh, nee, dat soe eigentlik, soe dat júst helpe moatte, omdat ast der gewicht op setst, dan moatte se wer tichterby komme. Mar, wat ik al sei, it giet foarnaamlik om de grutte bonke, dyn skeen, dy fangt it measte gewicht op.
Oké, en wat kin ik der no tsjin dwaan? Wat is de bêste metoade? Kin ik der medisinen foar krije, moat ik fysio, moat ik mear rinne kinne? Of wat moat ik dwaan?
No, wat we dwaan gean is as folget, we gean der even in foto fan meitsje, dat we sjen kinne, hoe stean dy bonken no tsjin elkoar oan. Stean se sa'n stik, stean se sa'n stik út elkoar, of sitte se sa al stikken? Om even, even om it dij oerdreaun út te lizzen. En sadree't wy dy foto ha, dan kinne we even sjen fan wat gean we no dwaan. It is, it is tink ik wol it gefal dat uh, der in operaasje komme moat, want as it gips net wurket, dan moatte wy in stap, in oare, in stap fierder gean.
Oh jee, no moat myn foet derôf, ik fiel it al. Myn ûnderbeen giet derôf, ik fiel it.
Nee. Wat ik wol freegje, jo ha noch wol in goed gefoel, in goed gefoel yn 'e teannen? Dan giet dat net gebeuren. Dat sil net gebeure.

Dat wurdt dan gewoan rjochte, dan gean we gewoan fia dy operaasje, gean wy dy bonken tsjin elkoar oan sette sadat se goed wer tsjin elkoar oan sitte en dat se goed oan elkoar groeie kinne. Want wat der faak, wat der by jo gebeurd is, dat hjit yn in medyske term, is dat in non-union. Dus it is gjin uny.

Se binne net by elkoar kaam.
Oké, no ja, dan moatte we dat mar dwaan.
No ja, dêr sille earst, we sille earst nei de foto sjen, wat dêr útkomt, en dan gean we, dan sil de ortopeed fierder gean fan wat gean wy dêrmei dwaan.

Nee, dat sil net gebeure.

Ja, no, dêr gean we net fanút. Dêr gean we mar net fanút.
It sil, we gean neat amputearje.

Dat sille we seker net dwaan. It is uh, oké. En ja, jo ha ek frege nei in trochferwizing, en wat ik al sei, wy gean dit sawiesa trochferwizen, want fjouwer moannen noch steeds net goed belêste kinne, dat is net, dat is yn de fierste fierte net normaal.

Want normaal is it fjouwer, seis wiken, is in normaal heelproses. En uh, wat ik ek al sei, jo ha wol diabetes, mar jo ha noch wol gewoan gefoel yn 'e teannen, dat betsjut dat de hiele trochblieding noch wol hielendal goed is dêr.

Oars is dêr toch ek wol in oplossing foar? Dan doch ik wol sa'n bionic foet derby.
Uh, dat kin, ja. In bionyske foet. Uh, ha jo fierder noch oare fragen?

Uh, no, uh, dat doar ik net mei hûndert prosint sekerheid te sizzen, want ja, der binne natuerlik wachtlisten en de artsen sille dêrnei sjen fan hoe wichtich dit is, allinnich dit gefal, dat it al hiel lang duorre hat, sille jo wol ik tink yn in wike wol holpen wurde. Sawiesa foar de foto's, dat we sjen kinne wat der oan 'e hân, en dat is foar jo ek fijn om te witten, wat der eksakt oan 'e hân is, no.
En jo witte it sels dan ek? Jo krije berjocht?
Ik krij berjocht fan de, fan de radiolooch en dan sil ik jo, dan sil ik kontakt opnimme mei jo om in nije ôfspraak te ha, en dan gean we even it hiele fierdere plan útlizze, wat de ferfolchstappen binne, wat de mooglikheden binne om it goed te litte helen.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

Jo ha derfoar leard.
Ha jo ek noch oare fragen?
Nee, nee, dat wie it wol.
Ja? No, hartstikke moai.
Moai.